Goeiemoarn, ik bin Johanna, ik bin wykferpleechkundige by de thússoarchorganisaasje wêr't jo jo oanmeld hawwe. Ik tocht ik kom even by jo del want ik hie begrepen dat, no ja, dat longkanker hawwe en dat jo eigentlik in bytsje yn de lêste levensfaze sitte. En ik hie ek begrepen dat jo noch wol in oantal fragen hienen oer it ien en it oar. Dus ik tocht, no even in petear.
No. Ik fyn it hartstikke fijn dat jo even lânskomme. It is natuerlik net niks, at je te hearren krije dat je net sa hiel lang te leven mear ha. Mar uh. Ja, ik, ja, ik ha it ynmiddels al twa jier, sis mar, ik ha twa jier longkanker. En uh. Ja, ik ha der mei leare leven, sis mar. En uh, no ja, no de lêste faze, dus uh. Dat is. It wie bot skrikken. Mar ja.
Want jo hawwe twa jier ferlyn hawwe jo de diagnoaze krigen, longkanker, en ik hie lêzen jo hawwe in pear gemotrajekten hân, mar jo binne no útbehannele. Ha jo op it stuit ek klachten? Ha jo, merke jo ek dat jo siik binne?
No, ik merk inderdaad wol dat it allegear wat minder wurdt. Dat ik, ik wurd wat koartamich, ik ha gelokkich noch gjin pine en dat wol ik eigentlik ek graach sa hâlde, dat ik gjin pine krij. Dus dat is foar my wol it belangrykste wat ik yn dizze lêste faze dan noch, wat ik dan net ha wol sis mar.
Nee, nee. Pine dat is ek wol ien fan de dingen, dy wolle we it leafst sa snel mooglik tsjingean, want pine is en net befoarderlik foar no ja foar de daaglikse leefomstannichheden. Hè, it belemmeret minsken fan it útfieren fan taken en hobby's dy't jo eventueel noch wol wat, hè, gelok bringe kinne. Mar it is ek foaral mentaal hiel swier at je pine hawwe. Dus dêrom binne we dêr ek wol hiel erch op rjochte om dat tsjin te gean. Mar dêr kin ik fierder wol letter op yngean. Want, hè, jo sizze ek jo binne wat koartamiger, no ik hie dan ek wol lêzen, hè dat komt ek foaral troch de tumor dy't der no sit. No sit. uh, dus gjin pine. Wat dogge jo no yn it daagliks libben? Hawwe jo no, hoe sjocht jo dei derút?
No, hoe sjocht myn dei derút. Ja, ja ik kin net hiel folle mear, dus ik merk dat ik wol oan it rinnen. ik ha wat minder enerzjy dan oars. No, en no, ik kom hjir aanst fan bêd ôf en dan probearje ik toch noch wol wat beskútsje te iten, of, en wat tee te drinken. En it leafst natuerlik mei myn frou, myn frou dy fynt dat natuerlik ek, dy hat it ek meikrigen natuerlik dat ik, dat it no sa is sa't it is. Is. en ja, en hoe sjocht myn dei der dan út. Ik, ja, ik skarrelje wat yn 'e tún om, ik ha noch in, wat beantsjes yn 'e tún en dat soart dingen, dus. No ja dêr kin ik dan wol aardich wol yn fernuverje.
Ja, okee, dat is wol fijn om te hearren dat jo dêr noch wol wat gelok yn fine kinne. Want hé, gekke fraach miskien, want it waskjen en oanklaaien, dat giet noch gewoan sels? Dat kinne jo sels dwaan?

En wêr helpt jo frou jo dan mei?
No, ik ha myn sokken dy kin ik wat minder oankrije, en no ja en ik kin net sa goed mear troch de knibbels, ja dat komt natuerlik ek omdat je wat âlder binne, en. Ja. Dus dat is wol lestich. En, no ja, it waskjen, no dat kin ik allegear, dat doch ik noch wol aardich.
No, dat kinne jo sels dwaan. Dat is wol hiel noflik om te hearren. En it iten, smakket it iten noch?
No, ik ha dus dy gemokueren hân, en dêrtroch is myn smaak wol wat, wol feroare. Kofje en sa, dat, nee dat is foar my, dat hoech ik net mear.

Moarns in bakje tee fyn ik lekker, stikje bôle, fleis makket my ek net echt hiel goed mear. Mar, fierder, ja je moatte toch wat iten ha. Dus uh, dus uh, mar en gelokkich kin ik noch sels ite.
Ja, ja want ja hè dat is natuerlik ek wer in oar ferhaal at je de foarke net mear beethâlde kinne of de leppel dan wurdt it ek alwer in hiel oar ferhaal, mar ik hear dat jo dat noch wol kinne.
Ja, dat giet hartstikke goed ja.
No ja, goed, en wat betreft medikaasje, ik hoech net krekt te witten wat jo slikke mar slikke jo al jo medikaasje noch? Of hat de húsarts ek sein no ja, we stoppe mei bepaalde pillen omdat uh, omdat at we sjogge nei it levenseinde dan hat it gewoan gjin nut mear om te slikken?
No, nee, nee, nee wy hawwe samen wol besletten fan no ja, sjoch it ôfskied natuerlik, mar ik, ja ik wol wol sa lang mooglik by myn frou bliuwe.

En alles wat levenverlengend is dat pak ik oan, ja. Want ja, we binne ek al hast sechstich, fivensechstich jier samen, dus dat is natuerlik wol, ja wol tryst eigentlik. Dus ik lit myn frou aanst wol achter, ja.
Ja, dat is ek, dat is ek ongelofelijk tryst, en dat is ek in hiel, no ja near foarútsicht, mar oan de oare kant, de rûte dêr nei ta hoecht net per se near te wêzen. Undanks dat jo wol ferstjerre kin, kin, kinne we rûte dêr nei ta noch wol sa ynrjochtsje dat jim dêr alle twa noch miskien rêst in in bepaalde mate fan sluting yn fine kinne. Mar dêrom sitte we hjir ek om dat in bytsje te bepraten want, hoe sjogge jo de kommende tiid eigentlik foar jo? Wat wolle jo noch graach kinne, wat, wêr, wat binne bepaalde eisen dy't jo hawwe?
No eisen, eisen ha ik net mear. Mar ja ik wol sa lang mooglik genietsje sis mar fan ús samen. En de bern en de lytsbern, dat, dat is foar my hartstikke belangryk. Om dat noch mei te meitsjen. Dat wol ik it leafst natuerlik sûnder pine dwaan en sûnder, ja, sûnder komplikaasjes, sis mar, ja. En it leafst bliuw ik thús wenjen, mar ja, it moat foar myn frou en myn bern ek net in soarch wurde dat se, dat se my aanst fersoargje moatte. En, dus, at it sa fier is en ik moat nei in fersoargingstehûs of in wit ik folle, dan, ja, dan is dat sa. Ik stean der eigentlik bêst wol hiel nochter yn.
No, dat is, op sich wol hiel fijn om te hearren, want ik hear soms ek wolris fan minsken dy sizze absolút net, ik wol en sil thús stjerre, dat is op sich hiel normaal om te sizzen. Sizzen, en dat is fierders ek net ferkeard, mar it is op sich wol moai om te witten dat jo dêrfoar iepen stean. No, at ik út erfaring sprekke kin is, hè, jo fiele jo no noch goed, jo dogge no noch de dingen dy't jo fijn fine om te dwaan, no ja, aanst sil dat op in stuit wol ôfnimme. Want de tumor sil wierskynlik wol groeie. Jo sille miskien ek wol tanimmend benaud wurde. No dan is it wol saak foar de thússoarch en foar de húsarts, dat wurdt wol wat in trijehoek, jo, de thússoarch en de húsarts, dan sille wy wol ôfprate moatte fan no hoe gean we no fierder. Ut erfaring wit ik dat bijvoorbeeld leechdrompelich morfine foarskreaun wurde kin tsjin de benaudens.
No dat is wol hiel goed. Want dat joech ik suver krekt ek al oan, ik sei, ik wol gjin pine hawwe.

En ik wol ek net as in kasplantsje sis mar wol ik dêr lizze. Dus dat wol ik ek net, nee.
Nee, no ja goed dêr ha je ek noch wer ferskate rûtes yn. No wat ik sis, hè, foar de pine en foar de benaudens dy foarkomme kinne, kin bijvoorbeeld morfine foarskreaun wurde. En net omdat, hè, dat de tumor yniens slinkt, mar jo hawwe minder, ja dat hjit dan ademhonger, en morfine dy nimt dat wat fuort. Dus jo sille wierskynlik wat minder benaud wurde. Mocht dat foarkomme. No, uh, sjoch úteinlik kin der, sjoch úteinlik komt it wierskynlik foardat jo bêdlegerich wurde. Dan kin derfoar keazen wurde om dat earst op te lossen mei bijvoorbeeld pleisters, morfinepleisters tsjin de pine en benaudens. Stel, jo dwale fierder ôf, hè jo gean noch fierder achterút en jo, jo falle yn wat mear, ja in soart ûnrêst. Dat sjogge je faak wol by minsken dy't, dy't no ja toch wol wat echt, echt oan it ein binne fan hun libben. Se wurde ûnrêstich, dus, uh, ja wêr moatte je dan oan tinke. Draaie, hiel folle draaie yn bêd, in hiele gekke grimas fan ûnrêst, dan kin derfoar keazen wurde om it palliatyf trajekt yn te gean en dan sjogge je wol faak dat der in morfinepomp en in pomp mei dormicum oansletten wurdt. En dan, dat sjogge je faak foar je at minsken echt stjerrende binne, dat je, hè, dat byld wat je miskien wol kenne fan bekenden, ûnrêstich yn bêd, yn sliep, en ien komt gewoan yn bêd te ferstjerren. Dat is net itselde as eutanasy, eutanasy is echt at je in middel krije dy't derfoar soarget dat jo dêrnei ferstjerre. Palliative sedaasje is dus echt mear it rêstich hâlde en it lichem jout it fansels op. Eutanasy is echt in middel tatsjinje dat jo deagean.
Ja. Ja ik ha al mei myn frou ha ik dit natuerlik ek al in bytsje bepraat al. En no ja ik ha wol oanjûn sis mar fan dat ik, ik wol net, of wy wolle net dat sy my sjogge lijen. Dus ik kies yn dat gefal, kies ik wol foar eutanasy.
Okee. No, dat is hiel dúdlik. Ha jo dat ek besprutsen mei de húsarts?

No, dat is wol noflik om te witten want, hè minsken, no helaas bestiet der faak wol de miskonsepsje dat, uh, ien wol eutanasy, dy jout it mei de húsarts en dan is dat regele. Wylst faaks giet der noch wol wat in langer proses oan foarôf, dus hè, meardere gesprekken. Mar it is al wol fijn dat de húsarts op de hichte is fan dat der in winsk is tot eutanasy. uh, no ja wat je dan faak sjogge is stel it wurdt op in gegeven momint ûndraachlik. Dan noadigje wy de húsarts wer foar út foar in petear, en dan wurdt der tegearre mei in scanarts, hjit dat dan, wurdt der sjoen fan, okee, no ja, is it daadwerkelijk ûndraachlik. Kinne wy niks dwaan om it lijen wat te ferljochtsjen. Dan sjogge je echt dat der eutanasy ek uh, no ja, dat dat tastien wurdt. Mar dat faaks yts foar in letter momint. We moatte earst noch nei dat momint tawurkje. En wat ik dan foaral hear is, ik wol gjin pine, en ik wol net benaud wêze.
Nee presys. Dat is foar my it alderbelangrykste, ja.
Wy kinne gewoan no de hús, hè, de thússoarch no ynskeakelje foar bijvoorbeeld, dat is hiel gek, foar it help mei de sokken yn de skuon. Dat is echt, dêr, sels dêrfoar kinne wy al delkomme. Dat.
Ja, ja. Mar, wy hawwe ek, wy hawwe it ek besprutsen en de bern dy, no ja, dy fine it ek wol uh, wol in dinkje natuerlik. Mar sa lang we ússels noch rêde kinne dogge we dat.

Want ik ha hiele leave bern en dy binne der ek altyd foar ús en dêr hawwe we it ek mei besprutsen en dy hawwe ek sein fan, sa lang oft wy heit helpe kinne dan helpe we. Ja, ja, ja.
No, dat is hiel dúdlik. Want wat we dan wol dogge is, hè, dat, we melde jo wol gewoan by ús oan yn 'e soarch, hè, jo stean gewoan yn ús systeem, mar op it stuit dat, en we sille dan ek wol kontakt hâlde, want op it stuit, no ja, dat de thússoarch seit fan ja goed, dit is gewoan net mear in ferantwurde situaasje, dan kin it wêze dat wy al wol yngripe. Mar ja, ik gean der in bytsje fan út dat jo en in frou en in bern hawwe dat dat noch net nedich is. Dan kinne we wol gewoan ôfprate dat we ien kear yn de safolle tiid even delkomme om te sjen hoe't it giet.
No dat soe ik wol, dat soe ik wol hiel fijn fine, ja, ja.
Ja. En dat we dan ek ôfprate kinne fan goh, is der ergens help by nedich, dus hè dat we wat, dat we it wat leechdrompelich hâlde en naarmate dat jo siker wurde dat wy mear yngripe en mear ynstappe.
Sjoch, uh, myn frou wit it ek allegear natuerlik, en dy sjocht oan my ek wol fan no it wurdt minder. En op in gegeven momint komt de thússoarch dy komt dan en dy sjocht dat dan natuerlik ek wol. En dy sil dan toch ek wol, wol wat faker komme nim ik oan.
Ja, ja seker ja.
Mar, dat sis ik, no ja ik, dat sis ik, dat ha ik al in pear kear sein, mar, mar ik fyn it wol belangryk dat ik sels gjin pine ha en dat myn frou en myn bern en myn lytsbern my net lijen sjogge. Dat fyn ik, dat is foar my it alderbelangrykste, ja.
Ja, no ja en dat lijen, dat is natuerlik in bytsje subjektyf, want hè, wat foar ien lijen is dat kin foar de oare helemaal gjin lijen wêze. Dus dêryn is it wol hiel belangryk dat we dêr helder oer yn petear bliuwe fan goh, hoe lûk, hè, hoe lûke jo it libben noch. Ek, lukt it noch. Fine jo dit noch draagzaam, fine jo dit noch leefbaar. Mar wederom, dat is ek dus ek wol in petear foar de húsarts, de thússoarch en jo. Omdat, hè, dêroer moatte je wol yn kontakt bliuwe meielkoar.
Want ik, want ja ik sil op in gegeven momint geestlik ek wol wat achterút gean natuerlik. En op in gegeven momint sil ik dat sels wol net mear, mear beslisse kinne. Nee.
Nee. Nee, no ja dy kâns bestiet, dat jo op in gegeven momint wat delirant wurde. Dat komt wol faak foar by minsken dy't dan echt uh, no ja terminaal binne dat op in gegeven momint dat de kanker bijvoorbeeld útsaaie kin nei de holle, of dat jo troch, troch de medikaasje gewoan verward reitsje. Ja, dat is, dat is yts wat, wat gebeure kin. Uh, no dêryn is it wol gewoan hiel dúdlik om ôfspraken te meitsjen en dêryn is it ek al wol hiel belangryk om uh, sjoch in húsarts mei gjin eutanasy jaan at jo verward binne.
Nee, mar goed dat jo dat oanjouwe, want ik ha dit, ja sjoch, ik bin natuerlik al twa jier lang bin ik siik en ik kom wol by de hûsarts. En dêr hawwe we dit ek dúdlik, dúdlik besprutsen. En ik ha, dêr hawwe we sels, dêr ha ik ek foar tekene sis mar. Myn frou wit derfan, myn bern witte derfan. Bern witte derfan, goed, goed dwaan. En at ik net mear sels, sels bewust bin om dingen oan te jaan, dan wit myn hûsarts fan no hy hat tekene en dan mei er dat, dat is toch sa? Dan mei hy toch dat.
Ja, dat sit krekt wat oars eigentlik, sjoch at ien verward is, sels al is derfoar tekene, mar at ien verward is, dan kin de húsarts hat weinich grûn, of der binne weinich húsartsen dy't dan sizze, ik tsjinje eutanasy ta. Dus dêrom sis ik, wy moatte goed yn kontakt bliuwe meielkoar, stel jo wurde no yts verward, okee, witst dêr is noch romte yn. Mar stel jo binne echt delirant, jo binne echt hiel verward wurden, dan is der gewoan net in húsarts dy't seit ja ik tsjinje no wol eutanasy ta. Dus wy moatte eigentlik dat momint al wat foar wêze, dat jo sizze no, ik merk eigentlik dat it steeds minder giet, ik merk dat ik, hè, dat jo frou ek seit fan ja goed ik merk ek dat myn man steeds verwarder wurdt, dan mei in húsarts noch wol eutanasy tatsjinje. Uh, mar ja goed dat is wat ik sis, hè, dat is de verwarring dy't der bestiet oer eutanasy, dat at derfoar tekene is, dat it dan wol mei. Mar dêr binne hiel, dêr giet noch in proses oan foarôf. En ien moat echt noch helder by geast wêze om sels te sizzen, ja, ik wol dat graach. Dus, dêrom bliuwe wy gewoan goed yn kontakt mei mekoar, hoe't jo it allegear erfare. En op it stuit dat jo sizze, no ik wit it net, dan, dan kinne we wat dwaan. Dan kinne we yngripe.
Dan pas kinne we yngripe. Ja.
No, yn it gefal dat dat momint al te let komt. En jo binne gewoan te verward. Dan moatte we it al hawwe oer, wolle jo dan wol palliatyf sedeard wurde. Hè, dat we jo dan oan de morfinepomp en oan in pomp mei sliepmiddel oanslute en dat jo dan gewoan rêstich sliepe.
No dat. Ja, dat wol ik wol ja.
Dat is uiterste, dat is yts wêr we leaver net oer neitinke wolle, we hawwe leaver dan eutanasy, mar stel, it gebeurt dat jo echt yn ien kear hiel verward wurde. Wolle jo dat dan wol?
Dan wol ik wol ja.
Ja. No ja, goed dat is dan yts ek, hè, dat is yts wat we dan faaks wat mear mei famylje dan ek ôfstimme, fan goh fine jim it goed dat we no in morfinepomp ôfslute en in dormicumpomp, dat sliepmiddel, no wat je dan sjogge is út erfaring wit ik, dat is net in lijdensweg. Dat is, dan sliepe jo gewoan. Jo hawwe gjin pine. Wy hâlde jo yn de gaten, no jo ha, jo hawwe gjin pine en jo sliepe. It is allinnich foar de omstanners is it soms wol wat, uh, no is it wat in oare erfaring fansels. Mar ja, goed, jo famylje wurdt wol gewoan belutsen yn ek dat proses. En hè, wat gebeurt der, hè. Hè, stel jo begjinne no gek te sykheljen, dan hoecht dat noch net per se te wêzen dat jo lije, mar dat kin gewoan in teken wêze dat jo oan it ferstjerren binne. Dat is yts, ja it ferstjerren, it lichem is dan krekt as in kompjûter, it lichem moat gewoan rêstich ôfslute kinne. En dêr hearre gewoan soms gelûden en bylden by, dy't wy as minsk net hiel fijn fine om te sjen. Mar wêr't jo as pasjint gjin lêst fan hawwe. Mar dat is yts wat jo faaks ek mei de famylje, wat ik dan miskien mei de famylje beprate moat at sy derby binne, fan goh hoe sjocht dat der dan út. Mar wy richte ús no earst yn, hè, de kommende tiid, ja eigentlik oan symptoombestrijding.

At jo benaud wurde dan gean we yn konklaaf mei de húsarts, goh kin der wat foar foarskreaun wurde, at jo benauder wurde kinne we sjen mei de húsarts, goh kin der wat foar foarskreaun wurde, en hoe, hoe lang kinne we jo noch fit hâlde totdat jo sizze it is klear.

Uh, no it soe yn prinsipe kin it wol mooglik wêze, ja hear.
Wat sis mar. Want ja, der binne ek wol sommige minsken dy gean nei in hospys ta. Ja.
Ja, kloppet. No, in hospys dêr wurdt foar keazen. At de thússoarch hiel dúdlik seit, de thússituaasje is eigentlik net mear wurkber foar ús of foar de famylje. Dus dat soe betsjutte dat jo, no ja, dat de famylje seit wy fine it echt te swier dat heit of myn man, dat hy noch thúswennet. Dat is te swier foar ús. Ús. dat kinne wy net oan. no. Dan faak sjogge je dat ien, of ien kin de, hè, famylje kin de, net mei de thússoarch de fjouwerentweintich oere soarch biede. Dan giet ien nei in hospys ta. Ta. of nei in elv-bêd. no. ELV-bêd. No, dat is yts wêr't jo foar iepenstean. Mar sa't it no liket, hoe't ik jo no sjoch, hoe't dat noch net. Jo hoege noch net nei in hopsys ta.

Ja no ja goed. dat, dêr stiet gjin ien op te wachtsjen. Is, uh, der binne weinich minsken dy't sizze no fijn, ik mei nei in hospys ta. Dus, uh, mar it is wol in opsje en it is ek net in hiele ferfelende opsje. It is net in uh, it is net it ein fan de wrâld at je dêr nei ta moatte. Hospises binne hiel faak gewoan ynrjochte op gewoan komfortsoarch, hè, wat wy dus ek bieden gean, dat is dus gewoan pynbestrijding, net ferlinge fan it lijen. Lijen, en sy helpe jo wêr't jo help nedich hawwe. Dus bygelyks at it allinnich mar mei waskjen en oanklaaien is en foar de rest rêde jo josels, prima. Dan is dat ek goed.

It is net it ein fan de wrâld. En it is seker wol it besjen en it betinke wurdich. Allinnich, wy kinne no ek earst ôfprate, we gean gewoan richten op soarch oan hûs sa lang dat noch kin.
Ja, dat ha ik it leafste ja.
Mei útsjoch op even no ja úteinlik eutanasy, mar mocht it no onverhoopt veranderd reitsje, stel jo sizze toch fan ik sjoch toch echt ôf fan eutanasy, ik wol sa lang dat ik kin noch libje en úteinlik miskien gewoan palliatyf sedeard wurde, en dan rêstich thús ferstjerre, is dat ek prima. Der is noch, it paad nei ferstjerren is hiel fleksibel. It is net, it is net in statysk yts. It is yts wat wy noch wol feroarje kinne.

Mar it is ek wol, saak om mei de famylje te bepraten wat wy ek as thússoarch wierskynlik wol dwaan moatte, kinne jim de soarch drage? Hè, lukt dat jim. Want dêr falt en stiet it in bytsje op.
Ja. Ja, mar dat is wol belangryk natuerlik. Dat sis ik, omdat ik hjir natuerlik al twa jier, ja al twa jier mei rin, hawwe we alles wol goed beprate kind. En sjoch dat is natuerlik wol hartstikke moai. En mar ja at it foar hun ek te swier wurdt, dan is der net in oare útwei natuerlik. Nee.
Nee, nee. Dus dêr falt en stiet it wol in bytsje op. Mar sa't ik it no hear, jo hawwe support fan de bern, jo hawwe support fan jo frou, no ja wy reitsje no ek betrokken en we hâlde mekoar dêrby ik tink gewoan oan de hân beet, en sadree dat jo sizze fan goh, ik ha toch echt mear help nedich en jo frou kin dat net biede, prima dan stappe wy yn, dan helpe wy jo wat mear.
Dat is hartstikke moai.
Ja. Dus jo ha yn dy sin hawwe jo gewoan wol in zeg oer jo eigen trajekt yn dy sin. Jo meie dat sels bepale. Uh, dan ha ik noch wol even in oar punt, dat is even yts foar ús administraasje, reanimaasje. Hawwe jo dêroer neitocht?
Ha oer reanimaasje. Uh. No ja, ik bin no yn sa'n stadium, dan sis ik fan no, it reanimearjen hoecht ek net mear. Nee, nee.
Nee. Nee, nee mar ja it soe dy, ja.

No ja, ja dat soe miskien. Ja, witst, ja. Ik ha dit ûnderwerp wol faker mei minsken besprutsen en dy sizze nee mar ik wol noch wol reanimearre wurde en dan moatte je it petear ha fan no ja tinke jo dat dat noch sin hat, mar dat is, bliid dat ik jo dat petear besparje mei.

It soe net it ein fan de wrâld wêze. Nee, nee. Der binne in hiel soad minsken en dy tekenje wol foar dy dea, gewoan net mear wekker.

Ja, dat is ek sa.
En ja, it is net oars.
Nee, nee, nee. No, ik tink dat jo dêr hiel nochter yn stean en ik tink dat ik dat ek wol beame kin. Dat is, ik tink net it ein fan de wrâld dat je net mear wekker wurde. Mar goed, dat betsjut noch net dat, dat we der aktyf foar wensen gean. Dan hawwe we dat, dat dogge we no ek wer net, we gean earst sjen hoe't it no rint. Want sa't, sa't jim, sa't ik jo no hear binne jo bêst noch wol, ûndanks dat jo siik binne bêst noch wol kontint binne mei jo libben. Ja. Fyn ik it ek skande at ik jo dat ôfnimme moat, dus, hè, we gean no earst gewoan rêstich fierder en we sjogge even nei de takomst. Ik tink ek dat it wol belangryk is dat, hè wy as wykferpleging wol yn konklaaf gean mei de húsarts oer de medikaasje dy't jo noch al slikke. Want, hè, stel jo wurde op in gegeven momint wol echt bêdlegerich, hoe sinfol is hertmedikaasje dan noch? Ja. Dat, net echt mear.

Dus. Mar dat is ek wat ik sis, dat is yts dat gean we gewoan stadichoan gean we dat bepraten. Ik ha ek wol kliïnten hân en dy ha tot oan de dea hun antydepressiva slikt want de húsarts sei no ja it soe no wol hiel sneu wurde at se dan en dea gean en dan ek noch depressyf binne. Dus, en dat is gewoan yts wat we gewoan stadichoan bepraten gean. En dêr belûke we jo by, dêr belûke we jo frou by en de famylje.

Mar jo hawwe dêr natuerlik wol de grutste zeg yn. Goed. Hienen jo dan ek noch fierdere fragen of dingen wêr't jo tsjinoan rûnen?
Uh, ja. Uh, no ja wy hawwe yn prinsipe hawwe we alles, alles hartstikke goed regele.

En tot, tot oant en mei de útfeart. En uh, en ik bin bliid dat ik dat, dy, dat wy dat noch samen dwaan kinne.

No ja, wat miskien noch wol fijn is foar jo frou of foar jo frou, is hè, jo komme op in gegeven momint te ferstjerren, en dan, dan binne jo der net mear. Mar dan bliuwt jo frou allinnich achter. Uh, ik wit dat by de húsartsepraktyk wêr't jo sitte, dat de geriatrysk, de geriatrysk ferleechkundige, dy dogge ek wol faak oan rousoarch. Dus hè, dat betsjut noch wol dat se even in kear delkomme, even om it petear, even om te freegjen hoe't it giet. Want wat je wol sjogge is by stellen wêrfan ien fan de twa komt te ferstjerren, ja dat de oar, dat it yn ien kear liket as oft de oar it allegear even net mear folhâlde kin. Dat ien yn ien kear net mear sa goed foar sich sels soargje kin en dan is it fijn foar jo frou dat we net allegear de hannen der fan ôf lûke mar dat der dan noch wol in koart lyntsje is tusken har en de húsarts. en miskien ek tusken ús. Dus stel, nei it ferstjerren, hè, alles is foarby, dan is it miskien wol fijn foar jo frou dat der noch wol even in professional delkomt.
Ik tink dat, ja ik tink dat dat, sjoch ik kin net, je har sprekke deroer. Mar uh, mar ik soe it sels wol hiel fijn fine.
Ja, no ja, ja.
Want ja, alle help dy't je krije kinne, dat is fantastysk.
Ja, nee nee, want dat sjogge we wol faak, dat nei it ferstjerren fan de partner, dat de húsarts noch wol even in pear kear delkomt om even de situaasje te polsen, mar ja goed dat is wol ek even yts wat we mei jo frou beprate moatte, fan ja, wolle jo dat wol, of dat jo frou seit fan, ik fyn it wol prima, dan hoecht it net.
Ja. Ja, miskien, miskien kinne we ek noch in kear tegearre komme? Dat it. Ja.
Ja, dat liket my in hiel goed plan. Ja, dat doch ik, ja dat doch ik ek wol faker.
Ja, dat soe ik, dat soe ik fijn fine en dat soe myn frou wol fijn fine tocht ik.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
No ja, goed, en fierders, ja, uh, even tinke, no ja de fraach dy't letter ek noch wolris by famylje opkomt, ja, wa moatte wy belje at, stel it is no sa dat, eutanasy, dat liket fan it paad ôf te reitsjen en jo wol, wurde wol palliatyf sedeard, no ja, wa moatte we dan belje at heit of man ferstoarn is. No ja dat soe dan bijvoorbeeld de eigen húsarts wêze at it oerdeis is, of de dokterswacht at it yn 'e nacht is. Uh, mar hawwe jo ek kontakt opnaam mei de útfeartfersekering dat jo terminaal binne en dat eutanasy of palliative sedaasje wol yts is wat deroan sit te kommen?

Nee. Dat soe ik al even dwaan, omdat, uh, dan kin de útfeartfersekering of no ja de boade. hè, jo moatte ôflein wurde at jo ferstoarn binne. It is fijn at de útfeartfersekering of de útfeartorganisaasje dêr't jo by sitte, dat dy dêr wol fan op de hichte is. Want dan kinne se dêr rekken mei hâlde yn hun tsjinsten. En dan kinne se dêr ek rekken mei hâlde yn it personiel dat se hawwe. No ja, dat is ek yts dat ha ik no ûndertusken ek wol leard, hè jo binne net de earste persoan dy't terminaal is mar ik ha wol heard fan útfeartorganisaasjes dat se dat wol noflik fine om te hearren fan goh, ik ha myn man, dy komt binnenkoart te ferstjerren.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 Hè, want wy binne natuerlik mar ien faset fan it ferstjerren, wy ha ek natuerlik de útfeart en dy hat der ek wol wat mei te krijen. Dus ik soe dêr wol even kontakt mei lizze fan goh, hawwe jim dingen wêr't wy op lette moatte. Moatte. wa moatte we belje. wat moatte. Wat moatte we dwaan. Mar dat.

Ja. En, no ja even om koart samen te vatten, jo fiele jo no noch goed, no dat is ek hiel fijn om te hearren. Wy hâlde gewoan kontakt, by pine of by benaudens dan nimme jo kontakt op mei ús. Wy kinne dan tegearre mei jo sjen nei goede medikaasje dêrfoar. Wy hâlde kontakt mei jo, de húsarts, mei jo en de húsarts oer hoe't it mei jo giet. Mochten jo no wol ferslechterje dan kinne jo, hè dan kinne wy gewoan ynstappe, dan kinne we gewoan ekstra soarch biede. En, it earste, no ja, ús doel, no ja, doel, dat klinkt ek wer sa krú, de wenssituatie soe wêze dat jo eutanasy krije. Litte we dêr dan earst ek gewoan rêstichoan nei ta wurkje. Litte we gewoan kontakt hâlde hoe't it mei jo giet, uh, hoe't jo it libben no noch erfare. En we moatte tink ik ynkoarten even mei jo en de bern en jo frou sitte oer hoe't it, hoe't it mei jo giet en hoe't sy it foar sich sjogge. Dus. No ja, litte we dat earst gewoan ôfprate. Uh, en jo moatte tink ik ek even dat petear hawwe mei jo frou fan goh, we moatte ek mei de thússoarch yn petear. Miskien hat jo frou ek noch wol fragen.
Ja, dat soe bêst kinne.
Ja, dat soe bêst kinne. Ja. Uh, hienen jo earst noch fragen? Of. Dingen dy't jo noch op it hert leine.
No ik fûn it yn ieder gefal in hiel fijn, fijn gesprek. En dêr bin ik hartstikke bliid mei. Mar op dit momint ha ik gjin fragen.
No. Litte we it petear dan no earst mar ôfslute, want it is ek bêst in hiel soad, dus it moat tink ik ek even bekomme en in plakje krije, wy hâlde kontakt, ik wachtsje even op jo telefoantsje fan wannear ik delkomme kin foar it petear mei de bern en mei jo frou, en dan beprate we dan wol wer even fierder hoe't it mei jo giet. Ik sil ek even mei, mei de húsarts belje dat wy no belutsen binne, sadat de húsarts ek wat ynformaasje mei ús diele kin. En dan hearre we wol wer fan mekoar, tink ik.
Dat dogge we.
No, dan fijne dei fierder.
Ja, selde. Tankewol.